Goeiedei.
Ja, twa wiken lyn bin ik wat siik wurden en ik ha wol goed rêst nommen, mar ik ha it idee dat it allinnich mar erger wurdt. No ja, ik ha wat pineholle en koarts. en no, ik ha it ek noch even mjitten en it wie hast njoggenentritich graden. En no ja, ik ha no pinekiel derby en ek, ja, it trochslikken docht my wat sear. En no ja, myn kiel wat opswollen en ik ha net echt, no ja, ik krij net myn enerzjy wer wat werom. Ik tink fan, no, even goed sliepe, dat sil my goed dwaan, mar dat, dat makket net safolle út. Ik bliuw in bytsje, nergens sin yn ha. En no ja, sels in slieppiltsje, ik tink fan no, ik moat noch even better sliepe, mar dat holp dus ek niks.
In slieppiltsje?

Hoe kaamst oan in slieppiltsje?
Ja, dat hiene myn âlders noch lizzen.

Ik tink fan, dy hienen sein fan dat wurket wol, mei goed sliepen. Hienen se in kear hân uh, by de fakânsje leau ik in kear yn it fleantúch. Mar no ja, ik bin sa net mear de âlde en ik bin no al in pear wiken thús en ik wol eigentlik wol wer oan 'e slach. Kinne jo wat mear fertelle?
Ja. No, we moatte earst mar ris even betinke fan wat der oan 'e hân is en dan sille we sjen oft we it ek oplosse kinne. Uh, want normaal oerdeis giest noch nei skoalle tink ik?
Ja, ik bin krekt mei in stúdzje begûn en ik woe graach oan 'e slach en it wie krekt nei de yntroduksje, wie it, ja, wie it mis.
Wie it mis.

Dat is net leuk, want ik tink fan ik kin júst, hè, krekt opnij begjinne en dan.
Ik soe krekt sizze, want oan it begjin fan in stúdzje past dat net fansels.
Nee, dêr ha ik hielendal gjin sin yn, mar goed, ja.
Hé, en do seist fan ik ha in seare, seare kiel. Uh, en uh, ite, lukt dat wol?
Uh, ja, wol aardich, ja. In bytsje, bytsje trochsette, mar net, it giet net sa, net sa noflik.
Net sa noflik, nee. En drinken, hoe giet dat?

Better as it iten, ja.

Hé, en do seist ik ha koarts hân, en hast no noch steeds koarts?
Ja, achtentritich punt sân seach ik op dat dinkje stean, dus wol in bytsje.
Ja. Uh, dus en nimst ek pynstillers?
Ja, in parasetamoltsje sa no en dan.
Sa no en dan, net struktureel?

En wannear hast foar it lêst in parasetamol hân?
Uh, ik tink justermiddei ofsa.

Even in piltsje deryn, oké. Sis mar, by in keelontsteking sizze we faak, seker as minsken echt in protte muoite mei it slikken ha, fan goh, nim even in oantal dagen struktureel parasetamol. Fjouwer kear deis twa, om echt in spegel op te bouwen, sadat dy pine goed ûnderdrukt wurdt, want it is, no drinkst wol goed hear, mar dat is mei name it belangrykste, datst goed drinken bliuwst, sadat dy kiel goed smard bliuwt. En dat we sis mar witte fan hé, ik drûgje net, net út, want dat moatte we net ha, dan krije we der gruttere problemen by. Hé, do seist, ik ha krekt de yntroduksjewike hân.

Ja, dat kinst wol sizze, ja.

Wie it leuk? Ik soe krekt sizze, wie it leuk? Moai, dat is fijn, mar no sitst hjirmei.
Ja, seker, ja. Ik hie ek noch in, ik hie in omke fan my, dy hie ek wat lêst seis wiken lyn fan deselde klachten en dy blykt dus de sykte fan Pfeiffer te hawwen, is dat net yts?
No, dêr sille we sa ris even nei sjen, goed datst dat seist, want sykte fan Pfeiffer, dat is seker wol besmetlik. Dus. En uh, no wurdt de sykte fan Pfeiffer, wurdt ek wol de kissing disease neamd. Do seist, in omke fan my, ja, ik hoopje net dat jim sis mar.

Mekoar op dy manier behannelje.
It is besmetlik dus.

Dus, mar it is foaral besmetlik fia speeksel, dus as je deselde toskeboarstel brûke, tútsje, uh, eventueel fia itselde beker drinke, soe kinne. Uh, mar dan moatst wol reedlik snel achter elkoar drinke want oars is it al opdrûge. Uh, hast ek pinebúk?

Ja, oké. Hé, en dochst ek oan sport?
Ja, seker.
Watfoar sport dochst?
Ik, normaal, wielrennen.
Wielrennen, oké. Hé, en rookst?
Uh, nee.
Nee. Uh, alkohol wol, ha ik krekt heard. Of net?
Ja, dat wie wol, sa't ik krekt sei, gesellich yn 'e yntroduksjewike.
Ja, dus oké.
En ek mei dat tútsjeboartsjen, dat soe ek wol kinne komme.

Uh, nee.
Nee, fijn. Goed. Ik wol even in pear dingen ûndersykje, omdatst seist fan hé, myn omke hie de sykte fan Pfeiffer. By de sykte fan Pfeiffer sjogge we wol faak dat it begjint mei in keelontsteking. Uh, mar dêr kinne de lever en de milt ek meidwaan, dus dat wol ik ek even ûndersykje. Dus ik wol graach even, yn 'e kiel sjen, even fiele, en dan gean we, de búk wol ik dus ek even ûndersykje, om nei de lever en de milt te fielen.
Oké, ja. Dogge we dat.
Goed, uh, no. Ik ha dyn kiel ûndersocht en dan sjoch ik inderdaad in pear dikke klieren. Uh, mar wat ik ek sjoch is in pear puntbloedinkjes, op dyn ferhemelte, en dat past echt by de sykte fan Pfeiffer.

Dus uh, ik tink datst wol yn in goede rjochting siest. Dêrneist hast yn 'e hals en yn 'e nekke allegear lymfeklieren dy't opset binne, dus ik ferwachtsje wol dat we dy kant op gean. No, ik ha ek field nei dyn lever en dyn milt, en dy binne op dit momint, fiel ik net dat dy fergrutte binne. Dus dat is fijn. Uh.

Dus dat, dat skeelt. No tink ik sis mar, it spilet sa'n twa wiken, datst noch yn 'e akute faze sitst. Uh, dat betekent dat dy búk miskien noch wol meidwaan kin. Uh, en uh.

Nee. It is sis mar, faak ast sjochst dat it begjin sa heftich is, dan knapt it ek wol reedlik gau wer op. Soms hast fan dy minsken en dy ha, no, trije dagen in bytsje keelontsteking hân en dy bliuwe dan wurch en wurch en wurch. En uh, dat knapt mar net op. Mar faak as it sis mar sa heftich yn it begjin is, sjochst ek dat it faak sneller wer, wer oer. Dus witst, dit kin wol in oantal wiken duorje, mar soms sjoch ik by Pfeiffer wol dat minsken echt in healjier wurch bliuwe. No, ik tink dat dat mei dy in slach tafalle sil. Uh, ik woe wol graach datst even bloedprikken giest, want dan kinne we namelijk oantoane datst de sykte fan Pfeiffer hast op dit momint. Uh, en dan prikke we ek even de leverwearden mei om te sjen fan hé, hat dy toch lêst fan dizze pfeiffer?

Uh, no, as ik it sa besjoch, dan tink ik, it kin hast net, net misse. Uh, en hoewol't ik de lever en de milt op dit momint net fiel, is it wol sa dat ik dy oanried om gjin kontaktsporten te dwaan. No is wielrennen net echt in kontaktsport.

Dus dat falt in slach ta. Mar witst, do moatst eigentlik gjin gekke dingen yn 'e búk krije. Dus bliuw foaral op 'e fyts sitten en fal dêr net, net fanôf soe ik sizze.
En kin ik myn trainingen wat opbouwe dan? Of hoe liket dat?
No, ik soe salang't ik sa wurch wie toch even rêstich oan dwaan. It is faak, yn dy akute faze, hoe mear rêst oftst nimst, hoe sneller it herstel dêrnei is.

Dus it is no even ferfelend, mar.
Ja, it sit ek net yn it aard fan it bistje. Dan tink ik trochpakke.
Ja, dat snap ik. Mar op de lange termyn, sis mar oer twa maand, dan, ast dy wer fit fielst, dan tinkst oh ja, it wie toch goed dat ik toen rêstich oan dien hie, want oars hie ik der no miskien noch yn sitten.

Oh ja.
Toch echt de kommende maand.
Oh ja. No, no ha ik der ek net echt sa'n sin yn, mar dat skeelt.
Nee, nee, mar ast dy sametien wer wat fitter fielst, doch echt even in maand gjin alkohol. We moatte, it firus moat eigentlik earst goed út dyn lichem wêze, want sa't ik sei, de lever kin meidwaan.

Uh, en alkohol en lever, sis mar alkohol wurdt yn 'e lever ôfbrutsen, dus as dyn lever wat oerstjoer is. No, dan A, dan hast miskien mar twa bierkes nedich om dronken te wurden. No, ik wit net wat dyn erfaring is, mar dronken wurde is noait myn doel sis mar. Sa noflik is dat net. Uh, en uh, de oare deis hast der ek in protte lêst fan, dus doch it gewoan even in maand net. Uh.
Even dissipline, hè?
Júst. Even no goed op dysels passe, sadatst oer in pear wiken wer fit bist en wer gewoan lekker dyn leven oppakke kinst.
En kwa, kwa stúdzje moat ik mar sjen wat lukt?
Ik soe krekt sizze, sjoch even hoe't it giet. Lústerje goed nei it lichem. Uh, besykje wat te dwaan uh, mar wol it op dit stuit mar heale dagen, ja, dan wurdt it heale dagen. Uh, en tink net no, hup, kop derfoar, trochsette. Dêr hast dysels allinnich mar mei te pakken.
Ik wol ek net fertraging oprinne, hè? Dus dat is.
Nee, fansels, nee, dat snap ik wol. Dus watfoar stúdzje dochst?
Ik doch kommunikaasje.

Tsjintwurdich kinne je oan it begjin wol kolleezjes online dwaan, ja.

Dat skeelt al in hiel ein, want dan hoechst net ergens hinne, dus dat skeelt al enerzjy, dus.
Mar de wurkgroep moat ik dan wol even ôfstimme, mar.
Ik soe krekt sizze. No, ast dat sa in bytsje, no sa't wy dat yn 'e genêskunde hybride neame sis mar, ast dat in bytsje hybride oanpakke kinst, dan.

It soe in moaie oplossing wêze. Ik meitsje noch even in formulier foar dy foar it bloedprikken.

Dus, en uh, dan, ast prikt hast, dan meist twa dagen letter sels even belje foar de útslach en dan gean ik derfan út dat it in befêstiging is fan in Pfeiffer. Komt der al wat oars út, dan moatte we dêrnei even in telefoanyske ôfspraak ha, want dan moatte we even sjen hoe dan, mar ik gean der eigentlik fanút datst in Pfeiffer hast. En dan is it gewoan in oantal wiken rêstich oan.

Nee. Dus ast in protte pine hast, meist inderdaad parasetamol nimme. En uh, goed, alle pynstillers dy't we ha, dy wurkje ek op de lever, dus by in protte pine mei it, mar sa weinich mooglik.
Oh, dus ek gjin antybioatika ofsa.
Nee, want de sykte fan Pfeiffer wurdt feroarsake troch in firus, it Epstein Barr firus, en tsjin firussen ha we gjin medisinen. Dus in antybioatika helpt net by in firus, dus ja, hoewol't ik dy graach natuerlik à la minút better meitsje wol, dat kin gewoan net.
Nee, no, geduld mar dan.
Helaas, ja.

No, dankjewol.
Sterkte dermei.